Foar jo dwaan.
Ja, no, uh, ik ha uh, in inkelplak. Uh, in moedervlek, op 'e rêch. En uh, ja, ik hie der oars net lêst fan, mar ik merk de lêste tiid dat hy toch wol in bytsje wat grutter wurden is. Is en no ja, ja, dus ik sit dan ek wol in bytsje wat sa te sjen sa fan en in bytsje wat te fielen. en hy fielt ek in bytsje wat rûch oan en hy jokket ek uh, ek faak. En no ja, ik sit ek te sjen oft der dan wol fan kleur feroaret, mar ja, dat kin ik net goed sjen. Mar. Mar ja, en soms dan bliedet er ek, mar dan tink ik ja, komt dat omdat ik der no oan oan it krabben bin, ja of nee? Mar dus ik tink, ik wol mar even sjen litte.
Ja. Nee, hiel goed dat jo komme, want moedervlekken binne altyd wol belangryk om even kontrolearje te litten. Ik ha noch in oantal fragen foardat jo út 'e klean gean. Uh, jo sizze no, dy moedervlek is grutter wurden, sinds wannear ha jo murken dat er grutter wurden is?
Ja, god. No, folgens my wie dat it lêste ôfrûne healjier. Mar ja, ik sit ek net sa faak op myn rêch te sjen, dus ik kin net altiten helemaal goed sjen wannear oft dat gebeurt.
Nee, dat binne meastal de partners dy't.

Uh, de minsken dan nei it sprekoere stjoere. Mar sinds in healjier, en hoe lang sit dy moedervlek sels al?
No, folgens my al in jier of tsien.
Oh, dus dy sit der al wat langer.

Jo sjogge no, nei jo fjirtichste meie jo eigentlik gjin nije moedervlekken mear meitsje. Hè, dat is, dat is per definysje is dat in bezoekje oan de húsarts wurdich. Mar dizze sit der dus al wat langer, en hy bliedet soms, mar jo klauwe der ek oan, dus dat is even de fraach oft it spontaan gebeurt of.
Ja, no ja, op in bepaald momint, dan bist inderdaad ek wol, no ja, hoe âlder oftst wurdst, datst inderdaad dan soms ek moedervlekken dan ek wol kwaadaardich, dêr is yts oer, no ja, dat wolst natuerlik leaver ek net.
Nee, want binne jo dêr bang foar?
Ja, ja. Dat is natuerlik wol it earste dêr'tst oan tinkst.
Ja. En wêr tinke jo sels oan?
No ja, ik hoopje dat it allinnich mar is datst âlder wurdst en dat it dêrom in bytsje wat ferfoarmet, mar ja, ik bin natuerlik wol benaud foar dat it dan kanker wêze kin.
Ja, melanoom.

Uh, no, folgens my, even sjen, dan moat ik even neitinke. Us mem dy hie lêsten wol in pear plakjes, mar ja, by in omke. Mar dat binne dan inderdaad allegear wat fan dy ouderdomsvlekken dy't dan sa no en dan ek wol wat.
Oh ja, dat wie gjin kanker.

Of miskien in hûdkanker dy't sich net útsaait.
Ja, ja.

Ja, dêr moat ik toch ja op sizze, ja, ja.
Smarre jo jo no wol goed yn mei sinnebrân?

Ja.

Moai. No, dat is hiel goed. Uh.
Mar ja, dan is de rêch noch steeds lêstich.
Ja, presys. En ha jo uh, ek noch oare plakjes dy't jo sjen litte wolle of dy't feroare binne?

No, dan gean we mar even sjen. Uh, dan meie jo wol even de rêch bleat meitsje. No, ik screen even de hiele hûd, de foar- en de achterkant en dan sjoch ik ek nei ôfwikende plakjes. Hè, dat neame we dan in ugly. Sjoch ik oan 'e foarkant sjoch ik gjin rare dingen, op de achterkant, ja, ik sjoch it plakje dat jo bedoele. No, dan, wat ik sjoch is in brún plakje, in bytsje grimmig gevormd. No, ûngefear oardel sintimeter grut en ja, kinst sjen dat it iepen west hat, it is ek in bytsje oan it, ja, oan it etterjen. Uh, ik pak even in loep derby. Loep derop. Uh, ja, wat ik sjoch is toch wat gaos yn it byld. Ik sjoch wol wat reticulaire lijnen en wat pseudopodia, mar ja, ik fyn it der wol hiel ûnrêstich útsjen. It foldocht eigentlik wol oan de kritearia fan in melanoom.
En wat bedoelst mei ûnrêstich?
Ja, ûnrêstich, dat. Dat it wol foldocht oan de kritearia fan in melanoom en uh, we hantearje dan in A, B, C. No, dat wit ik allegear net mear út 'e holle trouwens, mar goed. Uh, it is grillig gevormd, it is grutter as in sintimeter. Ja, it ulcereert wat en uh, ja, ik sjoch eigentlik gjin dúdlike symmetryske patroanen deryn. Dus ik gean oerlizzen mei de dermatolooch, want ik wol dat jo hjoed noch sjoen wurde. No, dan belje ik de dermatolooch. Ja, mei húsarts, uh, ik ha. Ik ha hjir in pasjint en dy komt mei in fertocht plakje. Uh, dy sinds seis maand oan it groeien is en soms wat iepen giet en ik tink oan in melanoom, dus ik wol graach dat se hjoed sjoen wurdt. No, dat is maklik, jo meie, jo meie no nei it sikehûs. De dermatolooch ferwachtet jo, en dan gean se der even nei sjen. Sil ik ek noch neame, wat oare differinsjaaldiagnoazes? No. No, hè, dan meitsje ik der in oar plakje fan, dan is it wat readrôze. Uh, no. Uh, no, ik sjoch op 'e rêch in rôzeread plakje. En uh, no, ûnder de dermatoskoop sjoch ik it sticky fiber sign, wat betekent dat der in, ja, dat der hiele lytse fezels fan jo klean oan it plakken bliuwe. Uh, sintraal sjoch ik, sjoch ik wat ulcererend, in ulcererende kearn. Uh, de scherpe grens, ik sjoch wat bloedfetsjes. Ja, dat docht my toch tinken oan in basaalcelcarcinoom en dat is eigentlik troch sinneskea is dat ûntstien. Dat is in foarm fan hûdkanker dat net útsaait, dat hiel lokaal is. Is. dus dat kin ik no wol fuorthelje, as jo dat wolle.
Klinkt beide hiel erch. Want wat is no it ferskil tusken kwaadaardig en goedaardig?
Nee, in basaalcelcarcinoom is ek kwaadaardig, mar dat saait net út, dat bliuwt hiel lokaal. En dan hast dan it ferskil tusken superficieel verspreidende basaalcelcarcinoom, in nodulaire en in sprieterige. No, dit is in superficieel, dus dat is hiel oppervlakkig. Dat kinne we hiel moai mei ferdôving, dan snije we der eigentlik in ovaaltsje fuort mei romme marzje. Uh, en dan stjoer ik dat op foar PA en uh, dan is eigentlik as it fuort is, is it fuort. En dan is dat klear en dat saait ek net út, dus dat is yts dat we hiel faak sjogge mei minsken en foaral de âlderein, dy't froeger net safolle smarde mei sinnebrân, dy sjogge toch nei hun fjirtichste, dat dy hûd toch wat skea oprûn hat yn it DNA.
En sit der dan ferskil kwa kleur yn? Dat it iene dan, in melanoom dan donkerder fan kleur is en uh, dy oare dan krekt yts, dat readrôzige?
Ja, in basaalcelcarcinoom is eigentlik altyd wat rôzeread. Rôzeread en de melanoom kin uh, mei pigmint wêze. want ja, in melanoom is eigentlik ôflaat fan de melanocyten en dat binne de sellen dy't ús hûd kleur jouwe. En as we dan yn 'e sinne sitten ha en de measten sizze oh, wat fijn, ik bin sa brún wurden. Dat is eigentlik helemaal net goed, want dy melanocyten dy binne dan hiel hurd oan it wurk. Binne in soart paraplútsjes dy't sich útsette, wêrtroch't je dus brún wurde, mar dy binne hiel hurd oan it beskermjen, hè, de hûdsellen oan it beskermjen tsjin dna-feroaring. Uh, en dat kin soms dus liede tot de ûntwikkeling fan in melanoom en dan, hè, ha we de bekende donkere, swarte melanomen. Mar der binne ek melanomen, dy ha gjin pigmint en dat binne guon wêr't je hiel erch op lette moatte, want dy hawwe gjin kleur.

Dus dy herkenne je ek net sa snel as sadanich en dan, ja, dat binne toch plakjes dy't dan ek sokke klachten jaan kinne as jo ha, mar gjin kleur ha. Dus dan, it is wol goed om altyd alert te wêzen op alle plakjes op jo liif, as der wat feroaret, oan 'e bel lûke.
Oké. En it feit dat it no dan dus gewoan in melanoom is en ik nei de dermatolooch mei, betekent dat dan dat dit dan dus gewoan hûdkanker is? Is dat dan dus gewoan as, wat, moat ik my dan dus gewoan soargen meitsje?
Ik tink dat it hûdkanker is inderdaad en in melanoom, uh, betekent per definysje langduerige kontrôle, mar ik kin fanôf dit plak net sjen watfoar soart en hoe djip oft it sit, want it giet foaral ek om hoe djip oft it sit, dat neame se dan de Breslow-dikte. En dat komme se pas te witten as dy fuorthelle is. En uh, dat docht de dermatolooch. En dy snijt dan mei in hiele romme marzje en dan stjoere se dat op, dan wurde de sellen besjoen, ûnder in mikroskoop en dan gean se sjen hoe't it sich ferspraat hat en ôfhinklik dêrfan folget dan eventueel ferfolchûndersyk middels scans.

Uh, wat de dermatolooch aanst sizzen giet en wat dy aanst fynt.

Ja, dat is wat de dermatolooch mei jo besprekken giet.
Ja, oké. No, dan bin ik toch bliid dat ik west bin.
Ja. Ja, en dan is der noch in oar soart hûdkanker, dat is in plaveiselcelcarcinoom en ja, dat is faak ek in bytsje rôzeread, mar it is faak in hurde, wat mear in, ja, wat hurd yltfoarmich, yltachtich substânsje sit dêrop. Dus as jo wat hurde plakjes ha, dy't ek groeie, dan moatte jo ek fuortendalik oan 'e bel lûke, want dy moatte ek fuorthelle wurde.

No, sterkte by de dermatolooch.